Moat ik gewoan it gesprek no begjinne?
Ja hear, begjin it gesprek mar.

Wolkom.

Ja, no, ik bin fan 'e moarn wekker wurden mei bêst wol stevige pinebúk.

Dat uh, no, ik hie justerjûn al in bytsje pinebúk en doe tocht ik dêr net sa'n soad fan, mar it wie fan 'e moarn wol in stik mâler. En eigentlik ek wol net allinnich rjochtsûnder, mar ek dat ik it mear by myn navel, dêr docht it eigentlik ek wol sear.

Uh, fan 'e moarn uh, ha ik der ek fan spuid, sa siik fielde ik my eigentlik. En no ja, de rêst fan 'e dei ha ik eigentlik wat stilsitten op 'e bank en ik merkte wol, as ik rêstich sit, dat it allegear wat minder heftich fielt. Wat minder sear docht.
Bewege, dat is te folle tink ik al.
Ja, dat docht wol sear inderdaad.

Ja. As ik kuchelje moat ek.
Ja. Hoe bist hjir kaam?
Ik bin hjir kaam yn 'e auto.
En hoe gie dat, it autoriden?

Ek oars? Moast toen ek echt dyn búk beethâlde? datst tochtst fan oh, dit docht sear? Uh.

Ja, ja. En kinst wol wat rjochtop stean of hast echt sokyts fan ik gean leaver in bytsje foaroer?
No, ik strek my net graach, nee. Mar gewoan, no, rjochtop sitte, dat, dat wol krekt.
En hiest ek, hast dyn temperatuer ek opmjitten?
Ja, dat ha ik fan 'e moarn dien. Dat wie achtentritich punt ien.

Dus no, oan 'e waarme kant, mar net dat ik metien tocht uh.

Wat wetter, ja.
Muoilik binnen te hâlden.
En uh, de ûntlêsting, hoe sjocht dy derút?

Ja.

En wat ik sei, fan 'e moarn wie it wol echt wat mâler. Bin ek in bytsje licht yn 'e holle.
Dat snap ik, ja, ik sjoch it ek wol oan dy, datst net helemaal fit bist, nee. Uh, en uh, wat soe ik no noch mear freegje? Hast ek wat foar de pine naam?

Ja, dat helpt ek niks, nee, nee.
Nee, foardat ik hjirhinne gien bin, ha ik noch in diarreeremmer nommen. Omdat ik noch yn 'e auto moast.
Oh ja, natuerlik. Ja.

Ja, en it is ek net sa, sa as, om noch even op de ûntlêsting troch te gean, uh, komt dat normaliter wol elke dei? Of hast ek wolris in pear dagen dat it net wol?
Nee, normaal gewoan wol elke dei ien kear tink ik, twa.

Doch ik it gerdyn even ticht. Der is hjir in ûndersyksbank en dan uh, meist dyn broek ek wol even los dwaan. Uh, en dan, dan gean ik even wat fielen yn dyn búk en ik gean der ek ris even wat op drukke en dan lit ik it wer los en dan moat ik even sjen fan hoe'tst derop reagearrest, oft ik ek wat fiel yn 'e búk, of dat it allegear soepel is. Sil ek even mei de stetoskoop even lústerje.

Om te sjen fan goh, hear ik wat bysûnders oan dyn darmen? Ik wol ek even nei dyn longen lústerje, ik wol even, eigentlik even helemaal sjen hoe'tst derby sitst.
Ja, no, bêst.
Ik sil dyn temperatuer even opmjitte, even dyn bloeddruk even mjitte, dus dan ha we even it komplete plaatsje.
Ja, goed.
Ja? No, dat ha we no dien. Uh, ja, as ik dy sa sjoch, uh, no, ik sit wol wat te tinken, it koe wol wat in, uh, in blindedarmontsteking wêze, of appendisitis sa't we dat dan neame.

Hast dêr wolris fan heard?
Ja, no, dat klinkt frij heftich.

Ja, ja. Ja, uh, sjoch, en ik kin dat net sa fêststelle, op basis fan wat ik sjoch, dus ik woe dy even trochferwize nei it sikehûs, dat de sjirurch der even in beoardieling fan makket.
Oké. In sjirurch, moat it dan operearre wurde? Of?
Ja, dat hinget derfan ôf. Dy uh, dy sjirurch, dy sil dy in grut part fan de fragen stelle dy't ik dy no ek steld ha. Uh, en uh, ik tink ek dat dy wat bloed ôfnimme wol. Uh, en dy sil ek even in echo meitsje. Dus dan giet er even mei in echokop op dyn búk sjen hoe't it derút sjocht, en op basis dêrfan sil hy beslute fan is it no wol goed te operearjen of net.
Oké, dus it kin ek dat dat net nedich is
Nee, mar dat hinget helemaal fan wat derút komt ôf.

En omdat it soms wol, uh, akút wêze kin, wol ik wol datsto no, hè, ik meitsje no de trochferwizing nei it sikehûs, ja.

Uh, kin ik foar no dan ek noch wat tsjin de pine dwaan? Moat ik júst wol parasetamol slikke? Of better net?
Ja, parasetamol kin wol, en foar de rest even niks ite en drinke, want stel je voor dat we sizze fan uh, der wurdt operearre, dan is it net handich ast in folle búk hast.
Nee, oké. Tsjek. En uh, it, hoe komt sayts? Kin ik dêr ek yts oan dwaan, kin it komme troch wat ik iten ha? Of?
No, dat is hiel muoilik te sizzen. It kin troch in baktearje komme, it kin troch, troch wat ferstoppingen komme. Ja, eigentlik, it ûntstiet en wêrtroch, komme je faak net achter, as it mar wer ferholpen wurdt.
Dus net beslist myn eigen fout?
Nee. Nee hear, seker net, nee. Nee.
Is, komt sayts ek werom, as ik it no hân ha, dat ik it no, by wize fan, in healjier letter wer ha? Of?

No, bale.
Ja, seker. Hasto ek wol ferfier om nei uh?
Ja, ik bin hjir yn 'e auto, mar no.
Ik soe net autoride as ik dij wie.
Nee? Moat ik my even ophelje litte?
Ik fyn dy der wol siik út sjen, dus, en do seidest ek datst wat, wat duzelich wiest, dus.
Ja, ja, foaral fan 'e moarn inderdaad, ek nei it spuien. Ja.

Oké. No, dan belje ik dêr even ien foar.
Ja, ik stjoer no de ferwizing. Ik belje se ek even op, datst deroan komst. Dus dan kinst sa troch nei it Frisius MC.
Bêst genôch. No, dan wie dit it foar no tink ik.

Tankewol, ja.
En de sjirurch dy bringt my wol wer op 'e hichte fan wat der gebeuren giet.
Goed, moai.